No, ik sjoch, dit giet net sa noflik.
Nee, no, do kinst miskien al sjen wêr't de pine sit inderdaad.

Wat is der gebeurd?
No, fan 'e middei, sakrekt, by it fuotbaljen, gie it eigentlik hartstikke goed. We stienen mei trije nul foar en opiens uh, lei ik eigentlik op 'e grûn. Ik haw ôfgryslike pine. Hjirre by de foet inderdaad, ûnderyn. No, dat is ek helemaal dik wurden. Mar uh, ik wit net hoe't it kaam is en ik wit ek net wat ik dermei moat, mar ik kin der niks mear mei.

Dat idee haw ik net hân. It wie, no, ik soe fersnelle nei de oare kant fan it fjild en toen gie ik troch de ankel, hie ik it idee.
Ja, ja. Oh ja, no, ik wol him even besjen. En lukt it om de, ja, om de broek wat omheech te dwaan? Of om him, ja, wat omheech krij? Ja.
Bytsje, ja.
Uh, ik besjoch him earst even, want ik sjoch inderdaad, no, hy is behoarlik dik.
Ja. No, dat foel my ek metien op inderdaad.
Der sit echt in hiele fochtpûde omhinne. Hast it ek kuolle al, of noch net?
Uh, de trainer is wol nei my ta kaam inderdaad en, no, de earste help dy hat it besocht te kuoljen, mar dy wisten it ek net metien. Dy seinen, it kin meardere dingen wêze.

Eins net, nee, it docht allegear.
En de teannen, kinst dy noch bewege?
Ja, wol in bytsje.

Ek lêstich, nee.
Ja, dat docht wol sear.

No, ik merk wol dat it hjir op 'e ûnderbeen allegear wol pynlik is. Ik tink dat it bovenbeen, dat dat wol tafalt.
En hast faker sokke klachten hân of net?
Nee, ik bin wolris earder troch de ankel gien, mar uh, mar dat hat noch noait sa'n sear dien as no.
Nee, nee. Nee, ik sjoch it wol. Do kinst him helemaal net belêste, do kinst der eigentlik niks mei. Kinst der net op stean.

Nee, fandêr dat ik de krukken mei hie inderdaad.
Dus it sit wat yn dyn achillessine, tink ik. Uh, en.
Wat is dat, in sine?
In sine, dat is de pees.

En ik moat dij even foar foto's stjoere.

No gelyk mar even. Dus ik kin no in ferwizing meitsje uh, nei de röntgen by it Frisius MC. En dan moatte se even sjen en dan krij ik dêrnei de, de útslach werom. En as se tinke fan no, we moate hjir gelyk wat mei, dan wurdt it gelyk trochferwezen nei de spoedeisende help dêr.
Oké, want ôfskuord, dat klinkt wol asof der yts permanint stikken is dan ek.
Ja, ja. En ast dat hast, dan moatst yn it gips.

Dat hinget derfan ôf, fan wat se sjogge op de foto. Hiel faak kin it mei gips, mar soms ek net, en dan, mar dan moat de sjirurch, dy moat dat beoardielje.
Oké.

Uh, dêr moat ik no dus aanst nei ta dan.
Ja, ja. It is uh, uh, rûte sânensantich. Dus ik ha no al even in ferwizing makke. Uh, en ik, ik belje se sa even ast oankomst en dan kinst gelyk uh,
Strompelje, ja, sayts.
Is der ien by dy?

Meastal wol. Mar ja, it is, se moatte gewoan gelyk even sjen. En der sit ek al wat swolling yn sjoch ik, dêr moat toch, dêr is toch in sjirurch foar dy't dat besjen moat. En dy kin dat ek better, we moatte toch earst wat bylden meitsje.
Oké. Want wêr'tsto it no oer hast, dat is dus wat oars as in swypslach? Of it is net in lyts skuorke dan?

Dus heger. Mar dizze is wol, en mei swypslach kinne je faak toch noch wol dy foet bewege, kinne je der ek noch wol in bytsje op stean. Mar do kinst hjir helemaal net op stean, kinst him helemaal net belêste.

En hast ek al wat foar de pine naam?
Ik ha sakrekt parasetamol krigen, mar ik wit net oft dat dat wol wat úthellet.
Nee, nee. Ik tink dat se júst sa gau mooglik mar even sjen moatte wat der echt oan 'e hân is.
Ja, no, dan. Heel ferfelend inderdaad. Gean ik dy kant op. Dan sjogge we even.
Sterkte dermei.
Dankjewol.